Uh, myn frou sei froeger altyd, toen se noch leefde, fan dat binne leverplakjes, dat binne ôffalstoffen, no ja, dy moatte dêr in plakje fine.

No ja, goed, uh, dat ha ik altiten, myn hiele leven hân. Dat is uh. Mar doe lêsten, toen uh, waard ik dûst, en toen sei de suster tsjin my fan oh, der sitte wat rûge plakjes op 'e rêch.
Ja.
Ik sjoch natuerlik noait op myn rêch, want no, dêr haw ik gjin sicht op. En uh, no ja goed, dat sei se, en ik tink fan no, it sil wol. Mar in wike letter sei se it wer. En uh, no dan geane je ris foar de spegel stean, mar ja, op de rêch te sjen is ek net sa maklik.

Dus, en ik ha ek, ja, ik sjoch net alles mear goed. Dus ik tocht op in gegeven momint fan no, miskien moat ik mar even it spegeltsje ha fan wêr't ik mei skear dan, en op dy manier sa sjen. En, mar toen seach ik al wol, teminsten ja, ik tocht hé, dit sjocht der wol in bytsje read út. En uh, ja, it is sa fan ja, dêr tinke je dan oan en dan fiele je him ek.

En dan tinkst fan no, miskien ha ik der wol wat pine oan. No ja, toen prate ik mei buorfrou, en buorfrou sei tsjin my fan oh, dat is kanker. Oh, ik sei, hoesa is dat kanker?

Want uh, hoesa, ik, no ja goed. Se sei ja, ik haw wol lêzen fan nee, as minsken in soad bûten binne en jo binne in soad bûten west froeger, uh, no dan krije jo kanker as jo te folle yn 'e sinne west binne. Dus uh, ik soe mar gau ris even freegje fan wat it is. No ja, dêrom sit ik hjir by jo.
Ja, seker. Mar jo seinen krekt ek, der wienen noch in pear oare susters, dy hienen it alris in pear kear besjoen?

It fielt oars.
Ja, ik kin it sels net fiele, want it sit krekt hjirûnder sis mar. En uh, dus se seinen ek fan, it wie noch gielich.

No, dan soe ik it graach ek wol even besjen wolle.
Ja, no.

As jo dat dogge, dan.
Ja, sekers. No, ik sjoch inderdaad, op jo rêch is ja, al wat in, ja, in moederflekje, it is wat, wat readich.

Hè, want we meitsje soms ek wol uh, foto's. Dan sette we dat yn 'e kompjûter. Hè, dan kinne we dat eigentlik sjen fan goh, hoe seach it der ferline wike of ferline moanne út. Dus ik moat op basis eigentlik fan wat ik no sjoch, no ja, tot safier beoardielje sis mar. Uh, uh, hè, jo seinen krekt ek, buorfrou hie sein fan goh, it kin wol kanker wêze. Binne jo dêr ek fan skrokke? Of tinke jo dêr no ek gelyk oan?
Dat is wol sa, dat je dan tinke fan hé, as dat sa is, dan moat ik wol gau ris eventsjes nei de dokter ta.

In dermatolooch.
Hè, fan, om dêr ris hinne te gean, want ja, der binne in hiel soad minsken, fertelde sy, dy't dit ha, en as jo der op tiid by binne, dan kinne se wol wat dwaan. Mar as jo te let binne, ja, dan is it te let.

Nee, inderdaad. Mar we moatte gelyk ek net fan it, hè, sis mar fan it erchste út, útgean. Hè, wat ik foar jo betekenje kin, hè, want ik sjoch inderdaad ek wol dat it, no ja, krekt wat, no ja, miskien wat oars as oars is. Hè, en uh, ik bin natuerlik gjin dokter en gjin dermatolooch, dus as it kwaadaardig of net kwaadaardig is, kin ik uiteraard ek net sizze.

Hè, fan ik wit wol fan, hè, begjint in plakje grutter te wurden, wat yn kleur te feroarjen, ja, dat kin wol in teken wêze, hè, der is miskien wat mear oan 'e hân.
Ja. De buorfrou hie it der ek oer fan dat it dan bliedt, as it de kanker is, dat it wat, ja.
Dat soe, mar it hat by jo ek alris bliede?

Op 'e rêch inderdaad. Mar ien fan de susters hat net dus sein fan goh
Nee, nee, se ha net sein fan ik sjoch wat of der komt bloed út of wat dan ek. Fan uh, hè, dus ja. It is heechút dat ik no tink fan oh, ja, ik fiel it wolris wat en it docht miskien wolris wat pine, mar dat is it. Hè, want meastal, jo tinke deroan, dus ja, dan witte jo wol, as jo deroan tinke, dan fiele jo it.

Dat ja, dus dat is dat ik tink fan uh.
En jo hawwe ek wol in hoop froeger yn 'e sinne sitten?
No, sjoch, dat, dat wie wol sa. Mar mei de holle en mei de earms ek wol, mar ja, it shirt net út. Dus yn dy sin, ja, krekt sa'n wielrenner.

As ik dit omheech doch, dan is it hjir wyt.

En ik tink dan ek fan no ja, frjemd dat dat sis mar dan gebeure kin. Dat, mar goed, je wurde toch wat ûnrêstich of ûngerêst fan sayts, en ja, ja, sy hat ek yn 'e ferpleging sitten, dus ik tink ek fan no, dy hat der ek wat ideëboel by.

Ja, no, net dat ik sa wit. Want, even sjen, folgens mij, ik wit sa net fan oft it yn 'e famylje foarkaam is. Dat uh, nee. Nee. Mar goed, wat ik sei, dus it falt my ek wol wat yts fan dat it froeger, no ja, of minder bekend wie of wat dan ek. Mar froeger hearden we hjir noait wat oer, en no tsjintwurdich, no ja, wat ik sei, stiet blykber yn 'e krante en minsken wurde wat ûnrêstich as se wat sjogge of fiele.

En dêr wurd ik sels ek ûnrêstich fan, dus fandêr dat je ek tinke fan no, soe it wat wêze. Dat. Wat tinksto fan dy plakjes? Wat betsjut dat eins? Want ja, moedervlekken klinkt nochal los, mar is dat wat myn frou froeger sei fan levervlekken? Binne dat afvalstoffen dy't sis mar dêr opslein wurde? Of uh?
Nee, dêr kin ik jo eigentlik net in goed antwurd op jaan. Hè, echt, no ja, hè, jo komme no eigentlik mei de fraach mei met name it plakje op 'e, op 'e rêch.

Ik kin myn befiningen derby sette. Uh, dan sil toch earst, uh, hè, de húsarts sil dernei sjen moatte. Uh.
Want is dy ynkoarten wer ris hjir oan it hûs? Of uh?
Ja, hear, ja. Hè, wy ha freed, ha wy altiten artseronde, dus dêr skriuw ik it seker foar op.

Ik kin jo net belove oft de dokter uh, hè, want ja der kin soms wat tusken komme.

Dan is gelyk de foto bekend.

En dan soe it moaiste wêze dat de dokter even by jo lâns komt, hè, dy kin earst de foto beoardielje.

En dat dy dan ek nei jo ta komt.
Ja, en even sjocht fan wat.
En even sjocht.

Oké. Want kin hy dat ek? Of net?
Uh, ik, hè, ik wit net, dat net alle dokters dogge dat. Hè, jo moatte echt wol in spesjalist ouderengeneeskunde ha.
Ja oké, want ik bin wol, dat ik no tink fan ik wol it ek wol witte. Hè, fan op in gegeven momint.
Dat snap ik, ja.

Mar sjoch, dat soenen jo dan ek eigentlik mei de húsarts beprate kinne. As jo sizze fan goh, ik wol eins toch graach nei it sikehûs, hè, dan belâne je inderdaad by de dermatolooch. No ja, dy moat eigentlik opnij wer beoardielje.
Oké, dus dat duorret dan noch langer yn dit gefal.
Dat duorret inderdaad wat, hè, want dat hinget úteinlik ek wer fan 'e húsarts ôf, as er tinkt fan goh, uh, ja, hoe needsaaklik is it, uh, hè. Miskien tinkt er ek wol ja, ik wol eigentlik toch dat jo ûnder spoed, by wize fan sprekken, nei it sikehûs gean.
Ja, no ja, ik tink ik bin sânentachtich, ik tink ja, foar itselde jild tinkt er fan no, dy âld man, dy hat genôch koste, dus uh, lit him mar moai. Mar uh, hè, wat, no ja, dat kinne jo tinke, fan uh.
Hè, as jo fierder sis mar noch aardich sûn binne.

Ja, ik sit hjir wol, mar ja.
Hè, dan binne der bêst wol mooglikheden. En as dan de húsarts it net fertrout, of sels it net dwaan wol, dan uh, wit ik eigentlik wol seker dat jo trochferwezen wurde nei de dermatolooch.
Ja, ja. No, dat is op sich moai. Dat uh, ja.

No, dus om it frij te sizzen, is der kâns dat ik it ha.
Dan is de kâns grut, sa net, dan lûke jo ien fan de susters mar wer oan it jaske en uh, ja, dan dogge we opnij in poging.

Dat kin ik earst foar jo betekenje.

Dus ik wit net oft jo fierder noch fragen earst foar my ha.
Op it stuit net.

Dat uh, tankewol.

Ja.